Ja, op in gegeven momint hast, naait it der wol wat út by jim thús, en toen fertrouden de buorlju it ek net mear mei dy lytse poppe fan oardel jier.

Toen hiesto sa'n protte op en sy koenen dat net mear oansjen, sy ha dat oanmelden by veilig thuis en úteinlik hat dat derta laat dat dyn bern út hûs helle binne. En yn 'e regel wurdt der dan juridysk ek it nedige regele, want dat betsjut datsto net mear as mem de âlderlike macht hast, hè, do hiest it, dy heiten wienen al bûten byld, dus do wiest de voogd. Ik wit net oft der noch in voogd yn byld wie?

Allinnich do? Mar goed, toen is, binne, it âldste bern wie al út hûs pleatst en no it jongste bern ek noch. En hiesto toen, ja, ik nim oan, dat uh.
Ja, de voogdij leit no mominteel net by my, nee.
Nee, dy leit wierskynlik by buro jeugdsoarch.
Ja, kloppet.
En uh, dêr hat de rjochter ek in útspraak oer dien.

Hè, der binne rjochterlike, juridyske maatregelen.
Ja, kloppet.
En do soest, tink ik, graach wolle dat de voogdij wer by dy komt, mar, ja, der moat dan ek ien fan de kinderbescherming, dy moat dan ûndersyk dwaan en, no ja, eigentlik, dy freget dan fan alles, krekt sa't ik no by dy doch om te sjen fan is it mooglik dat der wer in situaasje by dy thúskomt, dat it feilich genôch is foar de bern om dêr op te groeien.

En uh, ja, dat binne bêst wol flinke
Ja, it binne pittige trajekten inderdaad, ja. En it is gewoan ek frjemd dat der dan, ja, terecht natuerlik, ik bedoel goed dat it der is, mar dat der ien sa mei dy meisjocht hoe'tst alles dochst.
Ja, dan hast in gezinsvoogd en dy moatst eigentlik, no ja, eigentlik doch ik no itselde, ik praat mei dy fan hoe'tst it allegear dochst en wat dyn, en ik probearje ek derop oan te stjoeren dat der by dy thús in feilige situaasje ûntstiet foar de bern om dêr op te groeien. En úteinlik skriuw ik dêr in rapport oer, ik moat ek in advys jaan, wat myn yndruk is, oft it no wol of net fertroud is. En de bernerjochter, dy nimt dat ek wer mei. As der, hè, om de twa jier, dan wurdt der opnij besjoen fan uh, moatte we trochgean mei de voogdijmaatregel of net, en uh, no ja, sa'n advys wat dan jûn wurdt, neidat der natuerlik faak mei dy praat is, dat waacht wol swier mei.
Ja, en is it dan ferstannich om dat sis mar op myn to do-list te setten as yts foar no? Of is dat echt no earst alles wer op 'e rit krije en se der dan by betrekke? Of is dit proses ek al hiel erch belangryk foar bijvoorbeeld sa'n útspraak?
No, uh, asto, hè, do hast no in hiele to do-list fan allegear dingen om dyn leven wer in positive wending te jaan, en uh, no ja, it begjint natuerlik by goede plannen en goede foarnimmens, mar dêrnei folgje de dieden as it goed is, hè.

Dan moatst it ek sjen litte.
Ja.
Dus uh, ast bijvoorbeeld in trajekt dien hast by de ferslavingssoarch en do hast in opname hân en do bist fan de middelen ôf, en do krijst begelieding fan ien, en do meldst dy oan foar in oplieding en do hast it earste jier derop sitten bijvoorbeeld, dan litst ek sjen datst der echt oan wurkest, hè.

Bytsje by bytsje.

No ja, en as gezinsvoogd kin ik dat natuerlik ek meinimme yn myn reportaazje, hè, oan de bernerjochter, dat dy sjocht fan der binne hiele positive ûntwikkelingen. Mar ja, dy wol wol even de sekerheid ha dat it ek net by wurden bliuwt, mar dat it ek ta dieden komt. Want we kinne se natuerlik op grûn fan watst no allegear ferteld hast.

Ja, seker.
Sa. En dan soe it moai wêze ast toch wer de voogdij weromkrije koest op in gegeven momint.
Ja, dat is inderdaad wol it doel. Ik tink dat dat, ja, dêr doch ik it foar. Ja.
Wat binne it, binne it famkes of jonkjes? Wat hasto?
Twa famkes.

Ja. Op myn fiventweintichste. No, wer tsien minuten fol.